Tankewol, goeiemiddei.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
Nee, ik, no, we ha in soad pine. Ik rin ek muoilik, dus uh, en ik haw eigentlik net in idee wat der mis is.
Wêr sit de pine?
Uh, ik haw it idee dat it, no, hjirûnder by de búk.

Rjochterkant, ja. Hast dat wolris faker hân?

En dat ha ik no net altyd, dus.
Want hast al ûntlêsting hân?

Dus dêrom tocht ik ek, no, dat sil wol by de pinebúk hearre.

Mar ik merk no toch echt wol in stekkende pine en ek neidat ik nei de wc west bin, hè, dus net dat it opluchting jout om dêrnei dan.
En wie dat, gie dat wat mei flagen? Dat it erger wurdt en wer ôfsakket? Of bliuwt it steeds itselde?
Ik ha foaral it idee dat it útmakket wat ik mei myn liif doch, dus uh, as ik no bewege of kuchelje moat of uh, djip ynademje, dan uh, dan fiel ik echt dy stekken.

Nee, foaral net útstrekke en no, beethâlde ha ik eigentlik noch net probearre. Ik probearje der safolle mooglik fan ôf te bliuwen.
Want ik seach ek in bytsje krom.

Rjochtop stean?
Nee, ik haw inderdaad it idee dat krom stean, no, krom stil sitte, dat dat it bêste wurket foar my op dit momint. Want oars bin ik der ek echt, no, oan mislik ta, dat ik der lêst fan ha.

Ja, ik ha al in pear kear spuid. Fan 'e moarn, uh, ha ik it ontbijt útspuid.

No, in protte gal ha ik it idee.

Mar dat komt miskien ek omdat ik dan, nei fan 'e moarn ha ik ek niks mear iten, dus no, middeis moast ik dan wer spuie, mar dan falt der ek niks út te spuien. Dus ja, giel.

Dy uh, it is wol brún, mar ek no, frij, hoe seist dat, frij slop. Frij uh.

Ja, tin, ja, nee, wol echt diarree. Ja, seker.

Nee, mar wol ljochtbrún. Dus uh, no. Ja.
En uh, hast de ôfrûne pear dagen ek wat oars iten as oars? Datst tinkst, ik bin út iten west, ik bin op in plak west, of?
Uh ja. Nee. Ik sit even nei te tinken. Gjin hiele rare dingen, we binne trije dagen lyn nei de woksinees west. No, bin ik ek wolris in kear siik fan west, mar dan ek mear spuie as wat ik no ha.
Oké. Gjin pine toen, nee, oké.

No, ik wol even wat ûndersyk dwaan. Ik wol dyn temperatuer even opmjitte. Wol ik sels ek even dwaan, hè
Ja, dat hie ik thús ek al dien, it, ja, wie ek wer yts heger, ja.

Oké, ja.
Ik sil dyn bloeddruk even mjitte. No, dy is in bytsje ferhege, mar dat past ek wol as jo pine hawwe, dan giet je bloeddruk ek omheech en dan giet je hertslach ek omheech. Uh, ik uh, wol even dyn búk besjen en ik wol der ek even wat ûndersyk nei dwaan. Dus ik gean even mei de stetoskoop even lústerje nei dyn darmen.

Om te sjen oft ik ek bepaalde gelûden hear. Uh, ik wol ek even nei dyn longen lústerje. Dus do meist dyn boppeklean even útdwaan en dan meist uh, even goed ynademje en wer útademje in pear kear. Want dan kin ik oan 'e foar- en achterkant lústerje om te sjen oft ik ek wat frjemds oan dyn longen hear.

Uh, no, dan meist no wol even gean lizzen en dan gean ik earst even wat fielen oan dyn búk, hè, ik ha al even sjoen. Ik sjoch der oan 'e bûtenkant niks geks oan.
Nee, no, dat hie ik sels ek net inderdaad.
Fiel mar even as ik wat fiel en ik sil it ek sa no en dan ris even yndrukke. En ik druk him no yn, en dan is it noch wol los.

Ja, seker.

Ja, links ha ik in protte minder lêst.
Ja, ja.

No, dan meist dyn klean wer oandwaan. Ik wol ek noch uh, even in fingerprikje by dy dwaan.

Oké, en makket it dan noch út dat ik fan 'e moarn wol parasetamol hân ha dêrfoar? Nee, nee, want parasetamol docht niks oan de ontstekingswaarden, parasetamol is echt in middel, en dat wurket al hiel goed, tsjin pine en tsjin koarts. Mar it helpt net tsjin, tsjin ontstekingen. Wurdt wol faak tocht, mar dat is net it gefal.
Nee, nee, dat idee hie ik sels ek, inderdaad.
No, en ik sjoch no oan 'e útslach fan it fingerprikje ek al dat it flink ferhege is. En uh, as ik dy sa sjoch en ik hear dy, dyn ferhaal, no, op basis ek fan it ûndersyk oan dyn búk, tink ik datsto in blindedarmontsteking hast, of hawwe kinst.

No, dêr skrik ik al in bytsje fan.

Ja, nee, dat ha we yn 'e famylje wolris hân.

Mar dat uh, wie frij onprettig toen.

Ja, no trije dagen dat ik wol echt pinebúk ha.
Ja, en it giet ek net fuort. Dus ik wol dy trochstjoere nei de spesjalist, nei de sjirurch. En uh, dan giet hy in echo dêrfoar meitsjen, om te sjen wat der oan 'e hân is.

No, hy moat dêr earst nei sjen, wat it is. Ja, en dan makket hy in beslissing. Mar it byld is der wol fan, dus bereid dy derop foar dat dat gebeure kin.

Uh, want sa kin it ek net. Mar hy moat earst wol even fierder ûndersyk dwaan.
Wat binne de opsjes dan? Do seidest, operearje is in opsje, mar as er net operearret, ja, wat soe dan it ferfolch wêze kinne?
No, as it, as hy echt ontstoken is, dan folget in operaasje, ja. Want oars kinst ek hiel siik wurde, en ik wit net oftst dêr wolris fan heard hast, dat dy dan ek wol trochbrekke kin en datst dan allemaal ontstekingen yn dyn búk krijst. Dan wurdst eigentlik folle siker.

En sa'n, sa'n blindedarmontsteking, dat dogge se mei, dat neame se dan in laparoscopie, no, dan kinne se mei in, dan meitsje se trije gatsjes yn dyn búk.

En dan kinne sy sa de blinde darm derút helje.
Oké. Dus dy wurdt der dan echt helemaal úthelle? Ha ik dy dan nergens foar nedich?
Nee, it is in lyts stikje, dat hat eigentlik, ast him mist, dan merkst der niks fan. Uh, en it is ek sa, as jo dat no sa dogge, dan kinne se it mei sa'n operaasje dwaan. Mar asto der langer mei trochrinst en hy begjint, hy brekt troch, dan krijst folle mear ontstekingen. Ja, dan moatst oan de antybioatika, moatst miskien wol in gruttere operaasje dwaan. Dus it is saak om sa gau mooglik even te sjen wat der oan 'e hân is.
Ja, nee, dat begryp ik. Ja. No, bytsje spannend, mar ja.

Nee, ik bin hjir wol hinne riden hear, dus ja, ik bin net allinnich.

Oké, goed.
En op basis fan wat sy sizze, krij ik ek wer in brief werom en dan wit ik ek presys wat der, bin ik ek op 'e hichte.

Dankjewol.